Oké, no, hoi.
Goeiemoarn.
Hoi, goeiemoarn. Ja, ik bin hjir want, no, ik ha ekseem. Dat ha ik al altyd hân. Uh, en ik ha it foaral hiel slim oan 'e binnenkant fan myn earmtakken. Uh, mar ik merk de lêste twa wiken dat it echt slimmer wurden is, it jokket hiel bot, mear as normaal, it is wat reader, it is gewoan, ja, mear as normaal. En dat ha ik wol faker yn 'e wintertiid, dat it slimmer wurdt, mar ik ha it noch noait sa heftich hân.

Uh, ik ha, ja, der binne wol oare plakken inderdaad, bij de knibbels, dêr ek. Mar ik ha it altyd hjir echt it slimste hân, ik wit net wêrom't dat sa is. Dus ik ha it wol by oare plakken, op dit momint ha ik net echt in flare hân op oare plakken, mar allinnich echt yn 'e earmtakken.
Oké.
Ja. En ja, it is foaral echt de jokte. Ik probearje myn bêst om it net oan te reitsjen, ik wit inderdaad dat dat net goed is. Mar ja, soms ek foaral as ik sliep, dan ha ik it net troch dat ik it doch en ja, it wurdt gewoan heftiger.

Ja, dus ik freegje my ôf, wat soe it dan, is der yts spesifyk dat it, in reden dat it no sa heftich wurdt? En miskien is der in soart salve, salve om it, ja? Ja, wat is der mis mei, wat is der oan 'e hân.
Ja. Ik sil earst ris even sjen oft it inderdaad ek ekseem is. Dus mei ik it plak even besjen? Ja, ik sjoch, it is wol wat read. Dus fierders net dat it opsetten is of dat, ik sjoch gjin tekenen fan dat it ontstoken is, it is wol wat drûch en wat skulferich en dat drûge en skulferige is eigentlik wol hiel kenmerkend foar ekseem inderdaad. Dus ik bin it mei dy iens, dit is wol ekseem. Mar smarst der no ek al wat op?
Uh, ja. Ik brûk, ja, wat ik altyd brûkt ha sinds ik jong bin, uh, ik ken de namme net.
Nee, de lanettesalve?
Ja, dat is him. Inderdaad.

Dat brûk ik, ja, regelmatich as it echt, as ik it snel krij, dat it echt heftiger wurdt. Uh, mar ja, ik ha net yts oars probearre eigentlik, dat is altyd wat ik brûkt ha. En normaal wurket it reedlik goed, uh, ja.
Ja, want sjoch, ekseem is faak wol yts dat terugkerend is en watst it bêste dwaan kinst, dy lanettesalve, dat is eigentlik dyn basissalve. Want ik sjoch, hè, de rêst fan 'e hûd is ek wol wat drûch. En it belangrykste is, yn ieder gefal by ekseem, want ja, sa't ik sei, it is faak terugkerend, is datst de hûd goed fet hâldst. Hè dat, dus eigentlik foaral smarre, smarre, smarre. Dus dy lanettesalve, it is in fette salve. Dus dêr moatst eigentlik altyd mei ynsmarre en op it momint dat it even opflammet, hè, sa'tst seist, dy flare, dat dat wat komt, uh, dan moat it eigentlik toch wol mei in wat, no ja, antybioatika of swierdere salve mei steroïden deryn dien. Dat jouwe we it leafst net hiel faak, omdat dat wol de hûd wat tinner makket. Dus fandêr dat it ek belangryk is om ja, eigentlik as basis goed te smarren en goed fet te hâlden. En ja, dit is natuerlik al in hiel útgebreid plak, mar op it momint datst tinkst fan hé, ja dit flammet echt op, en ik kin it nei twa dagen smarren, hè, wat faker mei dy basissalve smarren, krij ik it net fuort, dan soe ik it dan fêst fuort yn 'e kym smoare om dan even ien kear in pear dagen toch even dy oare salve te brûken. Uh, om te foarkommen dat it ek wer sa grut wurdt.

Mar, uh, foaral is it ek belangryk om mei it dûsen, hè, moatst der even rekkening mei hâlde. Probearje, want ik wit net, bist alle dagen oan it dûsen? Of hoe vaak, ja?

Ja, want it dûsen is eigentlik, hè, by ekseem, ja dan soe dat wol wat minder faak meie, want dan hast in drûge hûd, dus it dûsen hat der ek effekt op. Ek hoe waarm oftst de kraan hast. Uh, ek kwa klean, hè, probearje safolle mooglik katoen, uh, side of bamboe te dwaan, uh, want, hè, sa as yn 'e winter, ast dan seist fan ik ha mear lêst, ja, ek ast wol draachst, kin it ek wat, hè, yn 'e winter kin it sawiesa wat erger wurde. Mar wol is bijvoorbeeld yts watst better net dwaan kinst, want dat fererget faak, it lokt ekseem faak wat út. Nee, ja, en waskpoeier, uh, ja, waskpoeier sûnder geur is faak wol goed om te, hè, om dat te brûken. Waskfersachter is net handich. En uh, ja, foar de rêst is it inderdaad foaral smarre, smarre, smarre. En foaral net krabbe, hè, mar ja, dat giet automatysk sa, hè.
Ja. Soe der ek yts, ja, ik wit net oft dat bestiet, mar soe der yts wêze dat ik der boppe-op dwaan kin om te soargjen dat ik net, uh, skrasse, skrabbe? Uh, foaral jûns bijvoorbeeld? Want soms ek, ik doch it automatysk, ik tink der net oer nei. Of no ja, ik wit net oft dat yts is.
Ja, it is toch it fet hâlden.

Oké. Ja. En soene der ek medisinen wêze foar uh, ja, gewoan tsjin de pine? Of is dat ek ferstannich om te dwaan? Of moat ik foaral fokusje echt op it smarren?
It is inderdaad foaral smarren. Der binne net echt medisinen tsjin de jokte. Der binne wol medisinen tsjin in allergy, mar ekseem is gjin allergy. Dus it is echt de hûd sels behannelje. Dus foaral, ja, fethâlde en op it momint dat it opflammet, dan toch even kortdurend dy oare krêm, mar wês dêr sunich mei.
Oké. En ja, in oare fraach dy't ik hie, is, ja, dit is net besmetlik, toch?
Nee, nee hear, nee. Hoechst net oeryn te sitten.
Oké. Uh, en ja, op de lange termyn, giet it altyd sa troch sis mar? Is der ek oait in momint dat ik derfan ôf komme kin? Dat ik net mear lêst ha fan ekseem?
Ik ferwachtsje dat it ekseem is dat it troch erflike oanleg is, want ik sjoch, do hast ek astma en bist bekend mei astma en heakoarts. En faak is dat toch wol dat dat toch yts erfliks is, dat dat toch wer iedere kear wer opflammet. 'e hûd sis mar. it komt toch iedere kear wer werom, dus it fet hâlden, dat is met name hiel belangryk. Uh, ast tinkst fan hé, dit begjint der wol oars út te sjen of dy sterkere salve helpt net, dan moatst altyd wer even oan 'e bel lûke. Seker ast seist fan no ja, dit sjocht der oars út, ik krij hiele koarsten derop, of wat dan ek, want dan kin it wol wêze dat der wat oars oan 'e hân is, sa as krentenbaard, hè, dan moat dat noch wer oars behannele wurde. Dus op it momint datst tinkst fan hé, ik herken dit plakje net, lûk dan even oan 'e bel, dan kinst ek altyd noch even in foto trochstjoere fia ús portaal. Kinne we dan op dy manier der ek even nei sjen.

En ik wol je toch noch even trochferwize nei thuisarts.nl, dêr stiet in hiel protte ynformaasje op. Uh, sil ik dy ek noch wol even in link fia it portaal fan trochstjoere, dan kinst yn dyn eigen tiid noch even neilêze. En mochtst dan noch fragen ha, dan kinst altyd even wer oan 'e bel lûke.